Ja, gean jim gong.
Oké. Uh, no, wolkom. Uh, goed om jo te sjen. Hoe is it?
Ja, no, ja, ik ha wat lêst fan it hert en ik bin dêr wat ûnseker oer. En uh, no, dus it sit my net helemaal lekker.
Nee, nee, ja, dat is ferfelend, hè, ek sjoen nei de skiednis dy't jo hawwe. Kinne je yts mear fertelle oer wêr't je lêst fan ha?

No, dat fielt net hiel fijn.

Nee, dat is net noflik. En uh, dy druk, dy pine, is dat altyd sa? Of as jo dwaan gean, bijvoorbeeld te fytsen of te rinnen? En is dat, hè, yts dat je dan foaral fernimme, of ek as je gewoan stilsitte yn 'e stoel?
Uh, dan moat ik even neitinke hear, hoe, wannear fiel ik it? Ja, ik tink dat it uh, ik fiel it ek wol as ik stilsit.

Dus it is net allinnich altyd by ynspanning, nee. Nee, dan fiel ik it ek wolris en dan is it ek wolris ûnrêstich.
Ja. En is dy pine der dan ek echt? Is it dan asof der in oaljefant op it boarst sit? Of mear in skerpe pine?
It is wol echt in oaljefant dan inderdaad.

En uh, binne der noch oare klachten dy't jo dêrby hawwe, neist de ûnregelmatige hartkloppingen sis mar en de druk op 'e boarst?
No, ik bin soms ek wol wat benaud.
Benaud, oké.

Ja. No, dan moat ik wat sneller ademje en dan no, dan wol it gewoan net.
Nee, nee presys. En uh, jo ha natuerlik earder stands krigen foar in hertynfarkt. Uh, ha se fêst ek wolris in hertfilmke makke, is dêr toen ek yts op sjoen? Of wie dat allegear goed? Of witte jo dat net?
No, dat soe ik echt net witte, nee. Wit wol dat dy plakkers ensa, dat wit ik, mar nee, fierder net, nee.
Fierder net. Oké. Uh, no, eigentlik tink ik dat it dan goed is om even sa de bloeddruk te mjitten. We ha noch in soart moai apparaat, in soart stôk, in metalen stôk, dy jou ik jo dan ek even, en dy kin dan sjen oft it hert regelmatich klopt, of dat der miskien in ûnregelmatichheid yn sit. Dus dat wol ik sa noch even dwaan. Uh, en ik bin even benijd, sitte der by jo yn 'e famylje fierder noch hertproblemen, hertproblematyk of hert- en faatsykten dy't foarkomme?

En foar de rest net, tink ik.
Wie dat dan ek by jim mem's kant, by minsken foardat se sechstich wiene? Dat se dêr lêst fan hienen?
Oeh, sommigen wol tink ik, ja, ja.

Uh, en ha jo op dit momint ek mear lêst fan stress, of oare dingen?
Dankjewol. No, ja, it is flak foar de fakânsje, dat is altyd even drok yn it ûnderwiis, dan moat alles noch klear en dan, mar ja, dat is elk jier sa.

Dat is dit jier eigentlik net oars as oars.
Net oars as oars, oké.

Uh, no, dan woe ik no graach even de bloeddruk mjitte. Dan doch ik de bân om, moatte jo even de earm rêstich op skoat hâlde. Net prate, dan pompje ik him op. Oké. Ja, dy is hûndertfivensechstich oer hûndert. Dat is wol in bytsje oan 'e hege kant. En uh, dan jou ik jo no dy stôk dêr't ik it earder oer hie.

Dat duorret even.
Sa fêsthâlde, tink ik.
Ja. Ja, mei beide hannen sa fêsthâlde en even rjocht stean bliuwe.
Ja. Miskien, oh, ik mocht net prate, hè, ûndertusken. Nee, sorry.
Ja, no moat dy opnij. Oké. Ja, dy wurdt net helemaal grien. Uh, ik tink dat it goed is as we dan toch ek noch even in hertfilmke meitsje, dat kin ik net dwaan, dat moat even by de dokter, mar dat kin hjir wol op de praktyk. Uh, en uh.

No ja, ik tink, miskien noch wol goed om noch even te fertellen.
Ja, nee, seker. En dat is, dat wie gewoan út it niks? Of ek nei bepaalde ynspanning? Of?
No ja, toen wie it ek wol wer wat oan it bûnzjen en wat ûnrêstich.

Ja, en wie der toen ek ien by jo? Of wiene jo helemaal allinnich?
Nee, der wie wol ien by my. Dy, ja, toen wie ik der ek samar wer.

Oké. Ja, want wêr ik in bytsje oan tink op dit momint is, hè, dat it miskien it hert dus, hè, wat jo ek fiele, net helemaal regelmjittich kloppet. Dat dy of in slach oerslacht of dat dy miskien, uh, de boezems fan it hert, dat dy wat ûnregelmatich oan it klopjen binne. En dat kinne we hiel moai sjen mei in hertfilmke.
Oké.

Ja, dat hinget der in bytsje fan ôf, fan wat we sjogge. Sjoch, we kinne hjir in hertfilmke meitsje en as we dat, hè, stel, we sjogge dêr wat op, in ôfwiking, dan ferwize we jo troch nei it sikehûs en dan gean se dêr fierder ûndersyk dwaan. Ik tink dat se dêr dan noch in kear in hertfilmke meitsjen gean.

Dat se dan prikke yn 'e pols?
Ja. Uh, en wierskynlik, hè, mocht it sa wêze dat der bijvoorbeeld boezemfibrillering is, dat se dan jo ynstellen gean op medikaasje en dat gebeurt dan faak, uh, dêr ûnder tasicht, sadat se it hertritme observearje kinne, krije jo in kastje foar, en dan kinne se sjen oft de medikaasje docht wat se wolle. Hoe heech oft de hertslach is, oft de hertslach ek daalt yn rêst, of dat dy miskien tidens it sliepen bijvoorbeeld ek net helemaal nei beneden giet.

Mar dat soe betekenje kinne dat ik dêr dan ek bliuwe moat dus?
Ja, dat soe kinne.

Ik ha gjin spul meinommen.
Dat doar ik net te sizzen.
No, uh, stap foar stap mar.
Dat is noch wol in pear stappen yn 'e takomst, hear. Mar uh.
Ja, oké. Want ik kin der sels net wat oan dwaan? Dat it sa giet?
Nee, dêr kinne jo echt niks oan dwaan. Nee, nee. Soms dan, dat hat te meitsjen mei de elektrisiteit yn it hert, en soms as minsken wat hân ha oan it hert, bijvoorbeeld in hertoanfal, dan hat it hert it wat dreger en dan kin it wêze dat dy wat op 'e hobbel giet. En soms dan, mei medisinen is it hiel goed ûnder kontrôle te krijen, as minsken it hiel ekstreem hawwe, kinne we ek soms in skok jaan, dat it hert wer yn it goede ritme sjit.

Oké. Nee, oké. Oké, dus hjir straks noch in hertfilmke en dan afhankelijk dêrfan fierder sjen oft der uh, wat der nedich is. Oft ik dan noch nei it sikehûs moat, of dat der yts mei medisinen of dat der niks komt, of. En sels miskien in skok of bliuwe, hear ik wol. No, ik hoopje dat dat meifalt.

En kin soks ek erflik wêze?
Ja, wat we witte, is dat as minsken foar hun sechstichste yts meimakke ha oan it hert, of faak, dat der dan in erflike komponint yn sit. No jo fertelden sels al dat it oan 'e memmekant ek foarkomt foar de sechtichste. Jo wiene ek jonger as sechstich de earste kear. Dus it kin bêst wêze dat dêr in stikje erflikheid yn sit, ja.
Oké. Oké. En hoe giet soks dan? Moat ik, ik ha trije bern, hè, dy binne ynmiddels, dy binne noch lang gjin sechstich gelokkich, mar no, moatte dy dan, wat kinne dy dêr, no, moatte dy ek in kear komme? Of hoe giet soks?
Ja. Ja, wat we kinne dwaan, is we ha by de húsarts in programma, it cardiovasculair risicomanagement. Uh, dêr kinne we ek even, hè, in ûndersyk dwaan, dogge we dan even in bloedûndersyk, foaral rjochte op golesterol, uh, we kinne even bloeddruk mjitte, even wat útfreegje oer de levenstyl en dat we dat even yn 'e gaten hâlde, want it kin bêst wêze dat bijvoorbeeld der in familiêre ôfwiking is yn it golesterol, wêrtroch't dat wat mear skade oan de faten opleveret. Uh, ja en belangryk om sûn te libjen. Dus uh, alkohol en roken te fermijden, genôch bewege, sûn ite, dat binne de dinkjes dêr't je sels in bytsje oan wurkje kinne.
Tsja, no ja. Dy ferjit ik leau ik mar even. As ik it goed begryp, moat ik dêrmei minderje, mar dat fyn ik lêstich. Mar ik hear wol, it soe wol ferstannich wêze as ik de bern ek even nei hun eigen húsarts stjoer.
Ja. Ja, dy kin ek even, hè, even foar de wissichheid, even in ûndersykje dwaan. En dan, ik tink dat it dan goed is dat se dan ien kear yn 'e safolle tiid wer even weromkomme om te sjen hoe't it dan is mei de bloedwaardes, as it allegear goed is, mar dat sil hun húsarts ek wol oanbefelje. Want ik hear jo yts sizzen oer dat lit ik even achter my, wat betreft it roken en alkohol. Kinne jo dêr yts mear oer fertelle?
Uh, no ja, ik rook noch graach. En uh, ja, in drankje fyn ik ek lekker.

Ja, en uh, jo sizze, ik rook. En hoe lang dogge jo dat al?
Ja, fanôf myn sechtjinde tink ik, toen bin ik begûn en no ja, ja, dêr bin ik altyd wat mei trochgien.
Ja, ja. En wat, roke jo sigaretten? Of sjek, of?
Sigaretten rook ik, ja.
Sigaretten. En hoefolle per dei ûngefear?
Ja, no ja, by in feestje is it wat mear, mar uh, no, wat sille we sizze. Fiif per dei? Seis per dei? Tink ik, ja, ja.

Nee, oké.
No ja, en as jo sizze dat dat ferbân hat mei myn klachten, no ja, dan moat ik it miskien dan toch nochris serieus overwege, mar ik tink wol dat it muoilik is.
Ja. En wat soe it sa muoilik foar jo meitsje?
No ja, it is sa'n gewoante, hè? It is wol gesellich en it is mei mekoar en ja, as je je ferfele, dan pakke je even in sigaretsje, ja.
Ja, ja, dat is dreech.
Ja, no ja, ja. Ja.
Ja, oké. En binne der ek foardielen dy't jo ynsjogge fan it stopjen miskien? Yts dat it jo miskien opleverje soe?
No ja, ja. As it kwa gesondheid better is, ja, ik wol fansels noch wol geniete fan myn bern en wa wit ris lytsbern en ja, dus ja, dat giet fansels wol, no ja, dat tink ik dan wer wol.

Ja, as dat dêr effekt op ha kin.
Ja. Ja. Ja, en is dat in ôfwaging dy't foar jo opwaacht tsjin de, hè, tsjin wêrom't je roken bliuwe soenen?
Ja, dat fyn ik wol in belangrike fansels. Mar ik wit net oft ik dat sa sels, witst, it is sa'n gewoante al jierrenlang, ja, hoe trochbrekke je dat? Dat fyn ik wol hiel lêstich, hear.
Ja, dat is ek dreech. Uh, wy kinne jo eventueel wol helpe mei begelieding by it stopjen mei roken en we ha ek eventueel uh, hè, hulpmiddelen of pleisters of medisinene dy't dêrby helpe kinne om te stopjen mei roken. Dus dat is yts wêr't je noch oer neitinke kinne, as je dat wolle.

Ja, seker. Ja.

Ja. Want hè, om werom te kommen op wat jo seinen oer kin ik sels wat dwaan, hè, dat soe wol echt in ding wêze, om te stopjen mei roken, dat hat altyd sin en dat is better foar it hert en bloeddruk.

Ik tink dat we al in hiel soad besprutsen ha. Stel, dat it no toch yts mei it hert is, wat net regelmatich slacht, wat kinne we dêr dan oan, wat is dan de mooglikheden?
Ja, uh, dan gean se it, grutte kâns, earst mei medisinen probearje. Faaks krije minsken dan, faak krije minsken dan digoxine, dat is in tabletsje dy't it ritme fan it hert wer goedmakket eigentlik en faak in tablet om de hertslach nei beneden te krijen, dus dan kinne je tinke oan yts fan metoprolol, misoprolol, uh. En dat regelje se yn it sikehûs. Wat soms sa is, is dat minsken net sa goed reagearje op de medisinen as dat we wolle soenen, dus dan bliuwt de hertslach toch wat heech. Dan kinne we bijvoorbeeld in skok tatsjinje om, hè, yn 'e hoop dat it hert sels it ritme wer oppakt, sa't it eigentlik normaal heart. Uh, en der is noch in operaasje dy't we dwaan kinne. Dat hjit in ablatie, dan helje se in stikje fan de boezem fan it hert fuort en dan hoopje se dêrmei ek dat de hertslach regelmatiger wurdt.

Soms giet it ek de oare kant op, dan reagearje minsken yts te goed op de medisinen. Dan giet it hert te langsum mei medisinen en te hurd sûnder. Uh, wat we dan noch dwaan kinne, is dat we jo wol medisinen jouwe en dat der dan in pacemaker ymplantearre wurdt. Dy soarget der dan foar dat it hert regelmatich bliuwt klopjen en net ûnder de fjirtich komt, bijvoorbeeld.

Ja, en dy pacemaker, want ik ha wolris heard dat, hè, dan ha minsken sa'n kastje en dy skokt dan eventueel ek, mar is dat wat je bedoele?
Nee, nee, dat is wat oars. Dat is in ICD, dy jouwe we minsken dy't in oare foarm fan in ritmestoarnis hawwe, dus dan soms binne minsken hiel jong en ha se in hertynfarkt krigen en dat komt omdat hun hert yn ventrikelfibrillaasje sjit, muoilik wurd, mar uh, dan, mei sa'n skok, kinne we soargje dat it hert wer yn sinusritme komt. En in pacemaker dy soarget derfoar dat as it hert net snel genôch giet, dus sadree't dy kard is, dat hy in ympuls jout oan it hert om toch in stroomstoot ôf te jaan om klopjen te bliuwen.

Ja, dat is in lytse yngryp. Dan krije jo in kastje ûnder de hûd hjir en der wurde trieden yn it hert setten. Dat ferskilt per persoan hoefolle, soms twa, soms trije. Uh, en dy meitsje ferbining mei de elektryske streamkes yn it hert eigentlik. Ja. Dus dan ha jo in, no, in yngryp fan ik tink twa oeren ofsa? En dan in revalidaasje mei de earm fan seis wike.

Oké, ik soe sizze, it is no fakânsje dus dan kinne se him fuort oanlizze. No bin ik der folgjend jier by de bern wer
Oh ja. Ja, dan is it goed glêd.
Ik wit net oft it sa snel giet, soks.
Uh, ja, hinget der in bytsje fanôf. As it, hè, as it moat, dan moat it, dus dan sille se dy snel ynplanne. It kin ek wêze dat it even in pear wike duorret foardat der plak is.
Ja, oké. No ja, ik hoopje dat it meifalt. Mar dit, no wit ik yn ieder gefal wat my miskien te wachtsjen stiet. Dat is wol fijn, om in bytsje foarbereid te wêzen.
Ja. Dus dan ha we it dêr even oer hân. Dan woe ik no graach it hertfilmke meitsje as, hè, en op basis dêrfan kinne jo troch nei it sikehûs of net. Krije jo wat kâlde spray. En uh, plak ik tolve dopkes op jo lichem.
Ja. Ik sil de klean wol even út ha moatte, tink.

Moat ik stil lizze tink, of net.

Even net te folle bewege, dan snapt er it net. Ja. Ik ha him hjir en ik lit it noch even oan de dokter sjen, mar.
Sjogge je der al wat op?

En dat betekent dat it net helemaal goed sit.
Ja, dat de boezems, hè, it hert hat boezems en keamers en dat de boezems eigentlik in bytsje sa dogge, yn plak fan tegearre knipe. Ja, en der komme hiel folle streamkes fan elektrisiteit en dêrtroch knypt dy net regelmatich en krijt de rest fan it hert folle mear en folle sneller ympulsen om te gean klopjen wêrtroch dat jo bêst dat fiele kinne, dy hertkloppingen.

En wat dûzelich, draaierich, min derfan wurde kinne.
Oké. No, dan bin ik hjir net foar niks dus, mar no ja.
Nee, hiel goed dat jo oan 'e bel lutsen hawwe. Ja.
Ja, ja. No, wachtsje ik it even ôf.